Want uh, no, ik ha al bêst wol lang faak pinebúk en in bêst wol folle jokte op allegear plakken. Uh, mei wat lytse útslach, uh, mar ik wit dus net wêrtroch't dat, wêrtroch't it komt en ik soe dat wol graach witte wolle.
Oké, en de húsarts, dy hat no in bloedûndersyk oanfrege om in oantal dingen út te sykjen?

Hast al faker bloedprikt?

Nee, noch noait, oké. No, prima. Wat we dan dogge, dan lis ik dy even op 'e ûndersyksbank, dan kinst even lizze. Hè, en dan hast ek minder kâns datst, hè, datst dy net hielendal goed fielst ofsa, hè, dus dat, dat is dan prettig om even te lizzen. En dan kinst dy ek better ûntspanne. Uh, ik helje, hè, bloed út de binnenkant fan 'e earmtakke, no, dat is dan samar gebeurd. It is mar ien prikje en it duorret mar hiel koart. Mei ik dyn earms even sjen? Ja, do hast hiele moaie bloedfaten, dus dat sil bêst wol yn ien kear lukke, hè, dat is helemaal gjin probleem.

Dus ik loads dy der gewoan trochhinne, gjin probleem.
Ik bin wolris by in, mei myn âlders mei west doe't se te bloedprikken giene en toen wie ik hjir yn deselde keamer en toen bin ik hast flaufallen.

Dus ik moat sizze dat ik der wol in bytsje bang foar bin.
No, datst op 'e bank leist, falt it oer it algemien mei. Dan, hè, de kâns datst flaufalle silst, dy is folle minder yn ieder gefal. En stel datst wol, hè, ast seist fan ik fiel my net sa lekker, dan kinst yn ieder gefal net falle. Hè, dus dan leist moai te plak sis mar en dan kinne we gewoan rêstich oan dwaan en dat komt allegear goed.

En kin it ek misgean?
No, sjoch, as minsken hiel muoilik te prikken binne, dan wol it wolris hiel lêstich wêze natuerlik en dat is dan ek logysk want dan moat ik ek sykje, hè, en ja, dan besikest natuerlik sa goed mooglik te prikken en soms giet dat dan wolris mis, mar do hast hiele moaie bloedfaten, dus ik, ja, ik ferwachtsje net dat dat by dy muoilik giet.

Giet hiel snel ferwachtsje ik.
En hoe faak en hoe folle moat der prikt wurde?
Uh, yn prinsipe, as it allinnich foar de allergy is, is it ien buiske. Dus dat is ek hiel snel, hè, dus ik gean even ien prikje mei in nuddeltsje en dan doch ik it buiske deroan, want as it prikje dien is, dan fielst der ek niks mear fan. Hè, dus dan, dan is it ferfelende ek gebeurd eigentlik en dan kin ik gewoan safolle buiskes ôfnimme as ik wol, sûnder datst dat eigentlik, no, hè, datst dat fernimst. Uh, mar by dy hoecht mar ien buiske, dus dat is ek snel klear. Ja.

Sille we begjinne?
Ja, dan moat it mar.
Ja? Oké. No, gean mar even lizzen. Ja. Doch ik earst even de stuwbân om 'e earm, want dan komme dyn bloedfaten moai nei boven. Dat nuddeltsje op it kokerke. No, even skjinmeitsje, fielt in bytsje kâld. No, ja, ja. Even drûgje. No, en wêr wennesto? Hjir yn 'e buert of net?

Ik kom út Ljouwert en ja.

Ik wurd wol in bytsje licht yn 'e holle.
Ja, no gewoan rêstich trochademje. Ja, no, buiske is al ôfnaam. Klear, ja. Watsje derop, helemaal goed.
No, dat foel ek wol ta.
No, foel ta toch?
Ja, dat foel ek wol wer ta.
Ja, presys. En hoe fielst dy no?
Ja, wol in bytsje licht.
Ja? No, meist noch krekt even lizzen bliuwe, helemaal goed. Ja, no, pleisterke derop, dat is helemaal klear. No, ien buiske. It giet fan 'e middei giet it nei it labaratoarium ta, der komt fan 'e middei in koerier. Dy hellet it op en dan wurdt it ûndersocht yn it labaratoarium fan 'e middei al. Mar goed, dit, dizze útslach duorret wol in bytsje langer. Mei allergyen is it altyd in bytsje langer de útslach, meastal in dei as fiif, sayts.

By gewoane reguliere dingen, dat is meastal de oare deis al bekend, mar dit duorret ytsje langer, ja.
Oké, en hoe fine se dat dan út? Wêr't ik allergysk foar bin?
Ja, se ûndersykje dat op allergenen. Dat binne de allergenen fan de dingen wêr't se ferwachtsje datsto allergysk foar bist. Hasto sels ienich idee wat it miskien wêze kin?

En ik kin ek net echt wat betinke wat ik no de ôfrûne jierren dien ha wêrtroch't it dan oars koe.
Nee. No ja, goed, hè, mei heakoarts is it natuerlik faak sa datsto mear ferkâldheidsklachten hast, hè, jokte yn 'e eagen, hè, prûste, hè, dat soart dingen. Uh, en jokte, ja, hûdútslach of pinebúk, dat soart dingen. Ja, dat wurdt dan faak wol wat mear relatearre oan dingen dy'tst ytst, hè. En no ja, dêr kinne se in oantal dingen fan útsykje. Uh, noch in spesifiker, ja, ûndersyk is uh, ja, troch hiele lytse prikjes yn 'e hûd te setten fan alderlei ferskilende allergenen. Uh, en dan kinne se sjen oft dêr, no ja, in reaksje op komt. Dat is noch in spesifikere útslach úteinlik. Mar it is handich om earst even ôf te wachtsjen wat hjir eventueel út komt. Hasto sels noch ienich idee wêr'tst miskien net oer kinst kwa iten? Hasto sels wat útsocht, of?
No ja, ik ha op ynternet wol lêzen dat it wol gluten wêze kin, uh, of bepaalde konservearringsmiddelen yn myn iten. Uh, mar ik ha mar net fierder te fier lêzen.
Nee, dat kin ek in hiel protte wêze, hear.
Ik kin mar better gewoan om in ûndersyk gean, want dan meitsje ik it mysels miskien makliker, as dat nedich is.

Ja, dus dat is, ein folgjende wike ofsa, soe dat dan wêze.

Dat fierder net, oké.

Ja, dus mei ûngefear fiif wurkdagen soe dat dan.
Ja, ja, presys.

En wat kin ik no yn 'e tuskentiid dan dwaan dat it, of kin ik dan niks dwaan?
No ja, do witst net wêr'tst gefoelich foar bist, hè, dus. Ja, soms is it sels handich om dingen in tiid fuort te litten, uh, bijvoorbeeld molke of no ja, ja, gluten, mar goed, dat binne bêst wol hiele heftige voedingswijzigingen eigentlik, hè, en dat is ek net sa datst it even twa dagen even fuortlitst en dan is it klear. Hè, dat binne toch faak dingen datst it sels útsykje wolst. Uh, foaral mei gluten bijvoorbeeld. Uh, ja, dan moatst bijvoorbeeld seis wiken helemaal gjin gluten binnenkrije en dan kinst pas sizze fan ja, it is wol of gjin.

En eigentlik moatst dêrnei wer in bytsje tafoege en dan kinst sjen fan hé, no krij ik toch wer deselde reaksje, dus ja, dan is der eigentlik de befêstiging fan hé, dat kinne gluten wêze.

Hè, uh.

Uh, ja, no, do kinst parasetamol nimme yn prinsipe.

Dat is yn 'e tuskentiid. Ja, de jokte, ja, no, dan de kuolsalve miskien. Want hast gjin iepen plakjes? It is mear gewoan wat reade bultsjes en jokte.

Ja, ja. Ja, dan kinst gewoan earst kuolsalve foar de jokte. Ja, en dan even de útslach ôfwachtsje fan it bloedûndersyk. Ja? En dan even sjen wat se dêrmei kinne.
En wat no as er út de test komt dat der eigentlik net echt wat dúdliks is? Dat der net echt yts is, dat der net echt út komt wêr't ik allergysk foar bin, sis mar.

Mar is it dan altyd sa dat it by in allergy, dat it út it bloed te sjen is?
Net altyd, nee.
Nee, dus dan komme der wer nije testen.
Net altyd, sjoch, as der wol wat út komt, dan witst it. Mar as der net yts út komt, ja, dan hast noch steeds fraachtekens fan wêr komme myn klachten wei, hè? Dus ja, dan moatte we fierder sjen. Dit is earst in stap tink ik, hè, wêr't se it dan besluten ha en ja, stap foar stap sjogge se fierder dan.

En uh, kin it ek wêze dat it in erflike allergy is? Bestiet dat?
Soe kinne, want do hast famylje dy't ek klachten hat? Voedingsintoleranties.

Uh, mar dy is der noait achter kaam wat it dan wie. Dus ja, ja, ik freegje my ôf oft dat itselde wêze kin miskien.
Dat is tink ik noch te faach om dêr konklúzjes út te lûken. Ja, ja. Sjoch, it kin wolris wêze dat ast echt meardere generaasjes hast dy't dat ha, hè, datst dan sizze kinst fan ja, do hast miskien wol mear kâns derop, ja.

Mar ja, as allinnich pake hast miskien dy't echt in bytsje deselde klachten hie, mar wat noait dúdlik wurden is wat it wie, ja, dan bliuwt it wol in grut fraachteken eigentlik noch.

Is prima. Goed.